No, goeiemiddei, ik sjoch dy ek wer even. Ik begriep fan 'e soarch dat it net sa lekker giet mei de parkinson, kloppet dat?
Nee, ik fyn it net leuk mear. Ik krij it net mear foar elkoar, it wurdt steeds minder, it lukt my net mear, it iten wol hast net mear. Ik sit fêst.
Jo sitte fêst.
Ik sit fêst.
En bedoele jo dan ek letterlik fêst, yn it dat je dan bijvoorbeeld even, hè, as jo stean gean, ek echt letterlik fêst steane?
No, it kin dus inderdaad dat ik it gewoan net mear foar elkoar krij te bewegen en ik wol it wol, mar myn lichem dy lústeret net mear nei myn gedachten. Dus it is gewoan ja, it lukt net, it lukt allegear net mear.
It lukt allegear net mear.
Ja, en al dy medisinen, it komt myn strôt út. Ik wurd der hiel.
It is in soad, hè, wat jo slikke moatte kwa medisinen, en it is faak op 'e dei. Hè, jo gean dan fiif kear deis, krije jo madopar en uh, dat is, dat is ek in soad, hè? Mar we kinne wol even sjen nei de dosearringen, want as ik jo sa hear, dan sizze jo fan goh, it sit, ik sit op bepaalde mominten fêst, hè, dan Uh, kinne jo fertelle welke mominten dat jo der lêst fan ha? Is dat moarns?
Moarns betiid meastal. Eigentlik en dat, dat duorret even, dêrnei dan wol it wol wer wat, mar.
En krije jo dan ek wolris in diskus, sa'n snelwerpende tablet derby? Op dy mominten?
Fan 'e soarch?

Uh, no ja, ik krij wolris ien, mar net, net standert.
Net standert moarns ofsa. Mar ik hear, jo binne ek net standert, fielt it sa stiif?

Och. No, sjoch, dan kinne we dat wolris even probearje, dat jo dêr in diskus foar krije. No, oars dan kinne se even teste oft dat in bytsje better wurdt dêrtroch. En hoe is it mei jo stimming? Want ik fyn jo der ek in bytsje somber by sitten. Kloppet dat?
No, it giet, ja, dy Parkinson wjerhâldt my gewoan om te dwaan wat ik wol, dus ik merk gewoan dat ik echt gewoan fêstsit mei, mei myn lichem en dat ik net mear bin sa as ik wie. En ik merk dat ik dêr gewoan hiel erch mei sit.

Wolris, wolris, mar net mear sa't it froeger altyd, ik gie altyd mei myn frou op fakânsje, no ja, dat wol ek al net mear en dan gean we noch wolris even deropút, ik bedoel, ja, dat wol hast ek net mear rollator en dan hast dy stoepen en dan, dat hâldt it ek allegear alwer tsjin, dus dan moatst alwer ergens hinne wêr't it allegear flak is. Hè, it is in hiele.
In hiele

Dus ja, it hâldt mar net op. Oeral binne wer obstakels dêr'tst oerhinne moatst en dan gean je wol de stêd yn, is it hartstikke drok en dan fielst dy toch net helemaal lekker dêr.
En ha jo dan ek lêst fan al dy prikkels om je hinne? Kinne je dat wat?
Uh, jawol. Ja, it is wol in soad hear, al dy prikkels ensa, dan moat ik my wol even wer, dat wurdt wol, no ja, dan moat ik even wer op mysels wer nei in tiidsje, dan moat ik even wer bykomme.
Hé, en hoe sliepe jo nachts?
No, ja, ik kin wol sliepe mar ik wurd wol in pear kear wekker en ik moat dan ek nei de wc, mar ja, dat wol hast ek wer net, dus ik ha no al sa'n flesse neist myn bêd, sadat ik net hieltyd derút hoech. Mar ik wol ek net myn frou hieltyd wekker meitsje, dus ik probearje wat rêstich, mar dat wol hast ek net.

Dat je soms, dat jo frou seit, oh, ik wurd skreeuwend wekker? Of?
Ja, no, se hat wol sein dat ik wat lêst hie, wat mear inderdaad, wat lêst fan ha en ik wurd sels ek, wit ik it dan net mear, want dan wurd ik gewoan wekker. Ja, ik ha der wol lêst fan inderdaad, mar ik wit der niks fan.
En ha jo ek lêst fan jo fuotten? As jo rêstich lizze?
Dat se.

Uh, no, dat falt noch wol wat mei.
Dat falt ta, oké. No ja, dus je sizze fan goh, ik ha steeds minder sin om wat te ûndernimmen, it kostet my steeds mear enerzjy.

En dêr sit ik gewoan hiel erch mei, want ik wol it wol graach, mar it wol net en ik kin it net en ik fiel my gewoan wat opsluten yn myn lichem, mar ek gewoan yn it ferpleechhûs, dat ik tink fan ik kin hjir gewoan net wei. It kostet, it kostet allegear in soad tiid en muoite, it is it gewoan net mear wurdich.
Nee, en soene je dêr ris oer prate wolle mei in geastlik fersoarger of in maatskiplik wurker? Oer de sin fan it leven, zingeving.
Ik tink wol dat it my kin helpe, mar ik tink dat it wol goed is foar, foar myn frou natuerlik, want oars sit sy ek altyd allinnich mar mei my en dan kin sy ek wol fan, wol foar in kear, as se even mei ien kin prate.

Nee, no, ik tink it, ik tink net dat ik depressyf bin, hear, mar it sjocht der gewoan even net sa posityf út mominteel, mar ik ha net rare gedachten oer mysels, yn dy sin sis mar.
Nee, dat is goed te hearren. En binne der ek, dat jo soms dingen sjogge dy't jo frou net sjogge? Bijvoorbeeld fûgeltsjes of minsken of?
No, ik hear wolris dingen en dan tink ik fan wie dat no ien dy't binnenkaam? Mar dan ha ik it tink ik yn 'e holle, dan is der helemaal gjinien, mar.
Dat beneame jo dan ek en dat beaamt jo frou dan? Of hoe wurket it?
Ja, no ik sei it altyd wol, oh, is hjir ien, dy bellet oan? En dan gie myn frou sjen, dan wie der helemaal gjinien. Dus op in gegeven momint tink ik, dan hat it ek gjin sin mear.
Ja, dat kin ek troch de Parkinson komme, hè, dat jo geheugen, jo brein der wat mei op 'e rin giet, dat dy dingen heart dy't der eins net binne.

Ja, it is in hiel yngewikkelde sykte, hè?